No, wat fijn datst hjir hjoed kommen bist om ris even yn gesprek te gean, want do woest graach wat mear witte, begryp ik, do hast wat in helpfraach thús. En uh, no, dêr woest graach in kear oer yn petear. Dus uh, no, ik fyn it fijn datst hjir bist en ik bin benijd hoe't it by jim thús giet.
Ja, no ja, it is op it heden nochal wat in soadsje, dus fandêr dat ik hjir even bin, want no ja, wy rinne der wat op fêst, dus ja, wat is de helpfraach, dêr probearje we, hè, dêr moatte we even achter sjen te kommen. Uh, hè, ús jonkje wolle we sa gewoan mooglik grutbringe en uh, no, safolle mooglik kennismeitsje litte mei it gewoane leven en wat it ynhâldt, mar ja, we binne ek noch oan it útsykjen wat binne syn beheiningen, is er, hè, hy hat it syndroom fan Down.
Ja, dat hie ik begrepen, ja.
En uh, no, hy is no ek gewoan noch hiel jong, dus ja, wat is yts wêr't we no wat mei moatte, en wat is yts foar letter? Uh, no ja, thús is it gewoan wol wat lêstich. Uh, hy is hiel bot lilk en uh, dus ja, wy witte net sa goed, dogge wy goed mei hoe't we it no dogge, en ja, ik rin der gewoan wat op fêst. Ik wit net, uh, oft ik him, ja, wêr't ik him no noch by helpe kin.
Nee, dat snap ik. En even foar myn byld, want hy is uh, hy is seis jier folgens my, lêsde ik, hè?

Ja. En uh, hy wennet gewoan thús. En hoe is de thússituaasje?

Ja, oké. Ja, dus hy is iennichst bern en do seist fan, no ja, we witte net oft we der goed oan dogge, want sa deistich mooglik opgroeie litte, en betekent dat ek dat hy op dit stuit nei in gewoane skoalle bijvoorbeeld giet? Of giet er nei in spesjaal plakje ergens?
Nee, we ha him no gewoan op in gewoane basisskoalle. Hè, tusken de bern út it eigen doarp ensa, want we tochten, no ja, dan sjogge we fansels wol wêr't it opút rint, oft hy, no ja, oft hy dan wol meikomme kin of net.
Ja, en yn welke groep sit er no?
Hy sit no yn groep twa.
Groep twa, oké. Dus hy sit noch wol aardich by leeftiidsgenoatsjes ek yn 'e klasse.
Ja, ja. Mar sjoch, hy moat aanst natuerlik nei groep trije en dan wurdt ek wol wat mear fan him frege en uh, no ja, skoalle dy seit fan, no, hè, hy moat dan miskien toch noch even groep twa noch in kear oerdwaan, omdat hy it allegear, no, wat langer uh, yn him omgean litte moat.

Mar ja, hy wol syn freontsjes ek net, hè, dêr hat er wol in goede klik mei. Uh, ja in pear berntsjes ek wer net, dus it is wol wat lêstich ek fan ja, is it dan, wêr leit it him oan? En uh, no ja, it is gewoan in bytsje yngewikkeld, want ik tink, no ja, lit him earst mar nei groep trije gean en dan sjogge we it wol, mar ja, wat ik sei, hy is ek wol hiel wurch en, no, soms bêst wol hiel lilk. Uh, ja.
Do seist, hy is bêst wol hiel lilk en wat, hoe ùteret er dat? Wat docht er dan?
No ja, thús foaral, hè, tsjin my sis mar, dan wurdt er hiel bot raze, en skoppe en slaan en eigentlik, ja, ik tink dat er gewoan hiel verdrietig is, mar ik wit it net sa goed sis mar. En om dat dan wer te stopjen en no, hy wurdt, ja, ûndanks dat er seis is, is it bêst wol in baaske, dus dat is wol, dat komt der wol echt op oan, ja.

Ja, ja. Hè, myn man, dy komt letter op 'e jûn pas thús út syn wurk wei, dus dy, ja, dan leit hy meastal al hast op bêd. Dus dat, ja, dy krijt dat net safolle mei, mar dat is, ja, fanút skoalle wei en dan uh, no, helemaal it jûnsskoft, dat is dan soms best wol even dreech trochkomme, ja.
Ja. En kinst dat sels noch in bytsje?
No ja, we sitte hjir net foar neat, fansels. Dus uh, dat is wol, ja, dat is wol lêstich. Ja.

En hy kin net echt it yn wurden bringe? Miskien, wat er, uh.
No ja, hy, hy kin wol prate, mar wol min, ja, hy hat wol wat in achterstân, hè, hy uh, kin noch net alle wurden goed fertelle en no ja, syn wurdskat is noch wol wat lytser as de measte bern fan syn leeftiid.
Ja, ja. Ha jim fierder ek alris, is der ek alris testen op bepaalde gebieten? Bijvoorbeeld uh, no ja, IQ-test-achtige dinkjes, of is dêr fierder noch helemaal net nei sjoen?
Nee, net in protte. Hè, we ha mear, dêrom seine we ek fan wy sjogge wol hoe't it aanst op skoalle rint en dan folgje we, dan wachtsje we dy advizen ôf.

Hè, fan ja, wêr dogge we no dan wol goed oan. Moatte we nei skoalle lústerje, uh, en him wol it jier oerdwaan litte, uh, of moatte we toch ergens oars noch nei sjen? Sjogge we dingen oer de holle? Uh, ja, wat is de reden wêrom oft hy docht sa't er docht? Ja, en miskien inderdaad wol in test dwaan.
Ja, en hy docht, merkst ek ferskil, stel, no, jim ha dan fakânsje, hat er dan ek noch steeds dat er sa lilk is? Of is it dan eigentlik wol wat gelijkmatiger? Merkst dêr ek ferskil yn, tusken skoalle en gewoane wykeinen?
Ja, no ja, skoaldagen freegje wol in protte. Mar ik tink dat dat foar elk bern fan seis wol, wol pittich is. Mar uh, ja, hy moat ek wol wat hurder wurkje natuerlik om it eigen te meitsjen, hè, wat se leare, dus ja, dat is foar my, klinkt dat hiel logysk, mar uh, ja, wy krije him tink ik wol yts rêstiger, hè, dan hat er gewoan minder prikkels en dan ha we gewoan, ja, oer it algemien dogge we in pear lytse útstapkes, mar dat is net in hiel soad.

Dus dan, merkst dan dus wol in bytsje ferskil, dat er dan wol wat minder, of dat er syn emoasjes miskien wat better ûnder kontrôle hâlde kin sis mar? Dat er wat minder lilk wurdt en dat er uh.
Ja, en dan is myn man der ek wat mear by en dy is ek bêst wol uh, no, dy ûndernimt dan ek wol in protte mei him, dus dan uh, ja, hè, dan binne se ek wol in protte even op paad tegearre, gewoan bûtendoar, en uh, dan doch ik thús gewoan ek even myn eigen ding. Mar uh, ja, dus dat is ek wolris wat wikseljend, mar oer it algemien binne de wykeinen wol aardich te oersjen sis mar.

Ja, mar troch de wyks is it echt wol, uh.

Ja, it is wol bikkelje.
Ja, nee, no, dat is inderdaad, en dat is ek wol pittich en dan komt it in soad op dij del troch de wike, dus ja, ik snap dat dat bêst lêstich is en dat der in hiel soad dingen spylje. En op skoalle, dêr ha jim dus wol al gesprekken hân, ek mei de learkrachten, en dy learkrachten, dy sizze dus allegear, as ik it goed begryp, fan no, lit him noch in jier groep twa dwaan.

En jim sizze eigentlik, kin er net leaver toch mei syn freontsjes mei nei groep trije.

Uh, dus uh, ja, dat is bêst in yngewikkelde fraach uh, natuerlik, want dat hat mei in hiel soad dingen te krijen, watst sels ek al oanjoust, uh, hè, hat der op skoalle ek alris in yntern begelieder meisjoen yn dit? Hat dy ek alris mei jim praat oer soksoarte saken? Of?
Nee, nee, dêr ha we it noch net sa oer hân, nee. Nee, it advys fan skoalle is, ja wat ik sis, mei name dus it jier oer dwaan en mar ja, hè, de berntsjes yn de groep ûnder him sis mar, binne ek in pear, en dy narje him hiel bot, dus dêrom bin ik der ek wol wat huverich foar. Dat ik tink fan dan hâldt er wol dat fertroude groepke sis mar. En uh, ja, ek om dan in bytsje te sjen fan no, wat, ja, yn hoefier uh, is it inderdaad goed om testen no echt troch te setten, hè.
En dat narjen, wat dogge se dan? En wêr hat it, no, hoe reagearret dyn soan dêrop?
Ja, dy snapt hiel faak ek grapkes net sa goed, mar dy bern dy, ja, dy ha wol, do sjochst ek natuerlik wol oan him dat hy it syndroom fan Down hat natuerlik en ja, dy bern, dy stekke dêr gewoan de draak wat mei. Dy uh, ja, dogge dêr gewoan wat flau oer, dy meitsje gesichten en dy slute him bûten, hè, en de pear, en der binne in pear berntsjes yn syn eigen groep en dy belûke him wol hiel bot derby, mar uh, ja, der binne wol in pear dy't him dan enoarm dwers sitte. En ja, dêr wurdt hy ek boas fan.

Nee, op skoalle dan giet er júst hiel bot yn sichsels dan, hè, dus dan ja, dan wurdt er boas, mar dan yn pleats, ja, thús giet er dan hiel bot slaan ensa, mar op skoalle dan giet er hiel bot, ja, dan giet er him ôfsûnderjen.
Dan giet er hiel bot wer werom yn himsels suver, as ik it goed begryp?

En krijt de juf dan noch wol kontakt mei him, of is dat dan ek uh?
Ja, no, dy seit ek dat se it hiel faak net meikrijt. Hè, it binne wol grutte groepen natuerlik tsjintwurdich. Dus uh, ja, dat is foar har lêstich te sinjalearjen, en uh, ja.
Want hoe grut is sa'n groep?

Ja, en binne der mear bern mei in spesjale, no, wêr't wat mear oandacht foar wêze moat? Of witst dat allegear net?

Nee, nee. Dus it is inderdaad, dus hy is wat dat oangiet wol in bytsje in útsûndering yn 'e klasse, mar wol hiel moai dat er gewoan op syn eigen basisskoalle yn it eigen doarp telâne kin natuerlik. Ja, dat is hartstikke moai. En uh, ja, ik tink ek dat it hiel moai is om te sjen, ja, yn hoefier oft dat past en oft dat kin, want dan is it wol hiel moai yn eigen omjouwing. Uh, mar ja, dan moatte je wol dy keuzes meitsje. bêst yngewikkeld. uh. Uh, en wat, wat soest wolle? Wat tinkst fan no, dat soe my helpe om dêr miskien ris mei ien dy't wat mear oer, no, it ûnderwiiskundige stikje, fan wat soe goed foar syn ûntwikkeling wêze? Of soest dêr ris mei prate wolle, oer dit stik, oer dit fraachstik? Want dit is natuerlik ien fan de dingen dy't, wêr'tst tsjinoan rinst, mar ik tink wol dat dit in belangrike fraach foar dy is, fan ja, hoe moat dat mei skoalle en wat no, wat is handich om te dwaan.
No ja, omdat de skoalle bêst wol, no, wat ik sei, yn it jier oerdwaan sitten bliuwt, wat hingjen bliuwt, en ja, we seinen dus earst fan skoalle is liedend, mar we sette sels toch wol wat fraachtekens der noch by. Dus ik tink dat dat wol in goed idee is, om dêr wat bemiddeling yn te krijen sis mar.
Ja, want no ja, dan soe der miskien ris ien mei jim meisjen kinne. Dy kin ek bêst ris in kear yn 'e klasse meisjen, fan hoe giet dat dan op skoalle, sadat der ek ris, no ja, ek ris even in blik fan bûten eigentlik ek even meisjocht, sadat de keuze net allinnich mar tusken skoalle en jim leit, mar dat der ek gewoan iemand oars ris even sjocht fan no, wat sjoch ik gebeuren? En wat sjoch ik yn 'e klasse ûntstean? En wat sjoch ik wat er docht? Dus no, dan.
Even in frisse blik ek, en ja.
En dan soene je dêrnei wer mei elkoar yn petear kinne om te sjen fan no ja, welke keuzes ha je, wat is wiisheid om te dwaan sis mar, uh, dus ja, dan kinne je op dy manier kinne je miskien better in ûnderboude keuze ek meitsje. Dus uh, want jim ha, ha jim ek al sjoen nei, want stel, even hiel plat sein, stel, hy kin no net op dizze skoalle úteinlik soe er dêr bliuwe kinne miskien, uh, op it gewoane, reguliere ûnderwiis. Ha jim ek alris om jim hinne oriïntearre oer wat de oare opsjes binne?
Uh, no, dêr ha we eigentlik earst noch net hiel bot nei sjoen. Uh, ja, ek omdat we gewoan, we seinen, omdat we, ja, as it safier is, dan sjogge we dêrnei.

Dus uh, ja, nee, as sa'n iemand tsjin ús seit fan no, jim moatte jim der even yn ferdjipje, dan doch ik dat seker.
Ja, dus dêr stean jim ek wol iepen foar, om te sjen, ja, as ik it goed begryp, tinke jim fan no ja, wy wolle gewoan it bêste, wat foar him it bêste is yn 'e ûntwikkeling.
Ja, seker en, hè, as dat yn it doarp kin en gewoan, wat ik sei, hè, binnen dy muorren sis mar, dan soe dat moai wêze. Mar ja, as it op in gegeven momint hiel heftich wurdt noch en it giet fan him ek in hiel protte freegjen, dan moatte je dwaan wat it bêste is en dan net, ja, dan is it miskien wat fierder fan 'e hûs, mar goed.
Ja, nee, mar dan tink ik dat dat wol goed is dat ik dêr gewoan in kollega fan my foar regelje, dat dy ris even kontakt mei jim opnimt en ek tegearre dan sjocht by skoalle fan no ja, wat binne de dingen wêr't tsjinoan rûn wurdt, ek fanút skoalle mar ek fanút jim, want ja, as hy lilk thúskomt, dat sjocht skoalle natuerlik wer net.
Nee, presys.
Dus uh, en oarsom, wat der op skoalle allegear gebeurt, dêr binne jim wer net by, dus it is tink ik hiel goed dat der gewoan ris even ien mei in frisse blik oan beide kanten sjocht.
Ja, en kin sa'n ien dan ek hânfetten jaan foar thús ensa? Foar as er dan, no ja, as hy dus sa'n lilke bui hat? Want no ja, ik kin him no tot sa fier noch hâlde, uh, ja, op in gegeven momint wurdst natuerlik ek wurch en, hè, hy wurdt aanst ek wer, hy wurdt aanst grutter, uh, no ja, en ik bin natuerlik ek mar gewoan syn mem. Hè, ik ha gjin idee fierder fan hoe en wat, dus, no ja, ik wit ek net oft dêr noch wat yn te beheljen is.
Ja, dêr is seker ek wol it ien en oar ek wol, ik tink dat de skoalle dan echt even ien dy't dat ûnderwiiskundige stikje ek wat mear wit sis mar dan echt ha moat, mar natuerlik binne der ek oare minsken dy't hiel goed ek witte fan no ja, wat jim dwaan kinne op it momint fan, no, toch krekt wat even tips en trúks fan, ja, stel, dit gebeurt en wat, no, wat kinst dan wol dwaan. Want ja, je kinne him no noch fysyk tsjinhâlde.

En as je it op in oare manier dwaan kinne, en der binne natuerlik wol manieren foar en dat binne heus gjin tovertrúkjes, it is net dat dat dan ynienen allegear, no, allegear oars giet, mar dat is wol, no ja, je kinne wol dingen oefenje en der binne ek wol minsken dy't dan inderdaad gewoan thúskomme, dy't mei jim meisjogge ek. Dus dat soe earst ek hiel moai wêze om in kear dan inderdaad nei skoalle op sa'n momint even mei te sjen, want ja, dan sjogge je ek fan wat der echt gebeurt.
Ja, want hè, dat is itselde as mei myn man, dy hat wykeins natuerlik in hiel oar bern mei, want ja, dan is hy folle rêstiger en no ja, as hy út wurk weikomt en, no, ik fertel him, no, ha se wer in hiel gefecht hân sis mar. En dan hat er sokyts fan no minske, wêr makkesto dy drok om? Dat hinderet toch niks? Hè, dus dat is ek wolris even, hè, dêrmei, hy sjocht ek net altyd wat der thús gebeurt foardat hy thúskomt. Hè, en dat is dan ek wol lêstich om him dat allegear goed út te lizzen.

Hè, want hy wol it wol begripe, mar as je it sels net sa fernimme.
Nee, nee, dan, as hy der net by is, nee.

Dan is it inderdaad wol even lêstich. En komme jim dêr tegearre wat út? En snapt hy dyn problematyk wol? Of?
No ja, it is no dus dat hy wykeins mei him ûnderweis, hè, bûtendoar foaral, want hy mei graach bûten boartsje, en no ja, myn man dy klust dan noch wat om 'e doar ensa, dus dan helpt hy syn heit wat, en dan kin ik gewoan even yn 'e hûs my wat deljaan en no ja, ek wolris even wat húshâlden ynhelje wat der lizzen bleaun is troch alle hektyk sis mar. Dus uh, no ja, hy snapt dan net altyd wêrom oft ik sa wurch bin, mar uh, ja, om dat soms goed út te lizzen en him dêr ek in goed byld fan te jaan. Jaan, ja, dat brekt my wolris wat by de hannen ôf sis mar. Ja, je binne jûns natuerlik útblust en dêr wurde je ek net geselliger fan, tink ek wolris fan no, feint, jou dy del.

No ja, tot safier. Mar inderdaad it stikje ynsicht, mei name foar him fanút myn eachpunt sis mar, dat soe tink ik ek wolris goed wêze, as ien uh, ja, dat miskien ris wat taljochtsje koe op in manier dat, ja, want ik krij it him net hielendal oan it ferstân. Hè, hy docht it omdat ik dat echt, no ja, omdat ik sis dat ik it nedich bin, mar hy hat eigentlik sokyts fan no ja.
Nee, want sjocht hy, want no ja, hy hat eigentlik dy boaze buien, dy makket hy eigentlik net safolle mei, begryp ik wol. Want yn 'e wykeinen dan uh, as er wat bûten omslaan kin mei syn heit, dan giet it eigentlik allegear wol.
Ja, dan is it bêst wol hiel rêstich en ja, dan is er jûns wolris, mar dat is net oars as in gewoan bern, dat dan even in bytsje hingerich wurdt en uh, dus dat, mar dat is net sa lilk as út skoalle wei, it is dan net, nee, dan wurdt er gewoan in bytsje gûlerich, mar dan is it net dat hy wer begjint te slaan en te

Hiel fysyk lilk wurdt, sis mar. Hè.

Ja, hy sei, no, as ik fyn dat dat nedich is, dan uh, dan moast ik dat foaral dwaan. Hy sei, mei skoalle, hè, mei name mei skoalle, dat stikje, dat snapt hy dan wol. Dat is bêst wol swart-wyt natuerlik. Mar uh, ja, mar ja, hy sei, dan, ja, sjoch mar wat der allegear is en wat helpe kin en uh, dêr docht er wol wat iepen yn sis mar, mar ek in bytsje omdat hy net sa goed wit uh, hoe en wat, tink ik, hè.
Nee, sa. Mar hy stiet der dus wol iepen foar? Want it is wol sa, as wy, as we thús ek dingen dogge, dan fine we it altyd wol hiel fijn as de âlders beide der ek by binne. Want uh, ja, dan kinne je ek mei elkoar in plan meitsje en dan, ja, it is gewoan wol hiel fijn as je dat mei elkoar ôfstimme kinne en dat iderien ek op deselde manier op in gegeven momint hannelet bijvoorbeeld, want it is tink ik ek foar jim soantsje hiel belangryk dat it gewoan hiel konsekwint eigentlik itselde dien wurdt troch beide âlders. En, dus dat is wol belangryk, dat hy dêr ek iepen foar stiet.
Ja. Ja, mar dat fierder ek wol, hè, dus as ik freegje fan, oft er dan in dei frijnimme moat foar sokke gesprekken of yts, dan sil er dat ek wol dwaan, hear, mar uh.
Oh, dus dat is wol.
Ja, ja, mar hy sei fan no ja, om sa earst even gewoan dit gesprek te fieren, hy sei, dat moast ik dan sels mar even dwaan.

Hy wol it wol begripe, mar dat, der rint toch ergens yts fêst sis mar.
Ja. En as je der net by binne, dat is ek altyd oars, dus dat is ek, dat is ek fanút him wol wer te begripen inderdaad.

Dus uh, nee, dat snap ik. Even sjen, ik uh. Ha jim wat, we hiene it niis natuerlik oer it gedrach, mar uh, hast ek, no ja, skoalle, want do hiest op in gegeven momint seist ek noch syn taalûntwikkeling, dat is ek noch wol in bytsje in ding, want hy kin wol wat wurden en hy kin, mar hy kin him noch net hiel goed uterje en hy mist ek noch wol wat, no, wat yn syn wurdskat.

Nee, want ik tocht ek, no, as hy nei groep trije giet, dan leare se ek mear wurdsjes ensa en ik tink, ja, dan rint dat wol los, tink ik. Hè, mei dat uh, artikulearjen en wurdsjes eigen meitsje en wurden snappe.

Want hy artikulearret, giet dat, want do seist krekt, artikulearjen dat leart er dan wol, mar is dat dan no noch wol, is dat lêstich foar him?
Ja, de R ensa en de L, dat is allegear wat, dat is wat gebrabbel sis mar.

Hè, dus uh, ja, dat is, mar ek dêr binne wol mear berntsjes yn 'e klasse dy't dat natuerlik ha, mar ja, fanwegen dat, dat syndroom, hat er wol dêr wat gauwer lêst fan ek. Mar uh, ja, nee, dat, ik tocht dat sil dan aansten miskien wol better wurde, as hy wat mear mentaal beuzich giet mei skoalle. Hè, dus uh.
En syn wurdskat op sich, fynst, fynst sels ek dat it ôfwykt fan ast nei freontsjes fan deselde leeftiid bijvoorbeeld sjochst? Of tinkst ek fan no ja, hy ken minder wurden? Of tinkst fan mwoah?
Ja, no, hy makket koarte sintsjes sis mar. Hè, en syn freontsjes, dy kinne wol wat mear fertelle en útlizze, of gewoan in folledige fraach stelle, hè, as dy ek by ús binne, dan kinne se by wize fan ek freegje fan no, meie we ek in snoepke ha, en hy freget dan allinnich snoepke.
Oh ja, ja. Hy koartet it wat yn.
Ja. Makket it, ja, en it is ek net dat hy it net wol, mar, want soms dan, as er ek oan it boartsjen is, dan hearst him ek wol wat brabbeljen, mar ja, nee, sa fier komt it tink ik gewoan noch net.
Nee, nee. Dat is, dus hy mist miskien toch wol noch wat yn 'e wurdskat ek, ja.

Mar dêr soe natuerlik sa'n ien dy't op skoalle meisjocht, sil dêr ek ongetwijfeld dat stikje ek meinimme, dat kinne we sowieso ek wol even ekstra derby sette, dat dêr ek even oandacht foar wêze moat. Want uh, dy ha dêr ek wol ferstân fan, om te sjen fan no ja, wat is gewoan en wat wykt dêrtroch wat ôf, want ja, miskien is it inderdaad gewoan wol dat er aanst noch wer wat fierder him ûntwikkelt, dat dat gewoan fansels wol komt.

En oars dan binne der ek wol wer manieren om dat inderdaad te dwaan, wat ekstra oandacht oan te besteden, no, logopedy is natuerlijk wierskynlik wol bijvoorbeeld.
Ja, ik soe sizze sayts sil dan wol derby komme.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

Ja. Dan hâld ik syn hannen fêst en, no ja, foar safier oft it my dan slagget, soms dan hâld ik him ek gewoan even sa hielendal tsjin my oan sis mar. En uh, no ja, dan probearret er noch wol sich los te wrikken en, hè, dêryn troch te gean, mar uh, nee, ik probearje him dan safolle mooglik gewoan echt, ja, toch beet te krijen en sûnder him, ja, sear te dwaan. Dat is net helemaal altyd onontkomelijk sis mar, want ja, se binne ek ferrekte snel noch.

Dus uh. Mar ja, dat besykje ik dan en, mar ja, dat moat dan soms wol meardere kearen achter elkoar want dan, no, hast him in bytsje rêstich en dan wolst it der even oer ha, fan hè, wat is der no, of no, soms moat er gûle. Uh, mar dan komt it dêrnei of healweis dat sa'n praatsje sis mar, komt it wer werom.

Dus dan bist bêst noch wol even in skoftsje ûnderweis, en of it duorret gewoan hiel lang foardat hy rêstich wurdt. Hè, en dan, ja, dus dat is bêst wol wat wikseljend. De iene kear dan is it mei fiif minuten is it klear, en de oare kear, no, dan bist echt wol uh, no, twa oeren, bist wol mei him ja. Op in en dan wer net en dan wer los en dan wer fêst. Ja.

Ja, earst hie ik sayts fan no ja, krekt as mei oare bern as dy it yn 'e kont sette, no ja, even op 'e trep en kuollest mar even ôf. Hè, samar ynienen begjinne te slaan en te goaien mei spul, dat dogge we hjir net.

Hè, en probearje út te lizzen en, mar ja, op in gegeven momint dan, dan fynst dêr ek gjin heil mear yn. Hè, hy snapt dat net.

En uh, no ja, dat is dan bêst wol wat frustrearjend en ek, no ja, op in gegeven momint, earst smyt er dan gewoan mei spul, mar hè, lang om let begûn er op in gegeven momint dus ek my te slaan en te skoppen. Toen tocht ik echt fan no moat it toch wol even oars, want dit is net uh, normaal. Dus uh, no ja, en de measte reaksje is dan natuerlik ek syn hannen beetkrije en no ja, wer útlizze fan hé, dat mei net, mar ja, hy is dan sa boas, dus dan heart hy dat ek allegear net.
Hast gjin kontakt mei him op it momint dat er sa lilk is.
Nee, nee. Dan is er gewoan helemaal, ja, suver bûten himsels.

Foar no wol, ja. Ik wit net hoe lang oft dat noch duorret. Mar uh, ja.

Ja, want it komt fysyk der dus noch, no ja, wol op oan sis mar.

Nee, nee, dat is, nee, net ideaal.
Nee, nee. Dat snap ik. Uh, even tinke hear. En uh, no ja, do seist niis noch, fan stel, op 'en doer in oare skoalle, dêr soene we wol oer neitinke wolle, en hoe sjochst dat sels fierder foar dy? Uh, ast nei him sjochst, fan hoe sjochst foar dy dat hy by jim grut wurdt, sis mar? Hast dêr sels ek wat in byld by? Of hoe?
Dy wolle wol hiel graach noch in broerke of suske foar him, no ja, krije, as dat kin. allinnich wy binne dus ek wol in bytsje, ja, we ha no dus al in jonkje mei it syndroom fan down en wy tochten, hoe't hy no, no ja, de hiele tiid de wike trochkomt sis mar, is it dan noch ferstannich om dat no te dwaan foar him? Uh, en foar ússels. Hè, ja, as we wer in berntsje krije mei in syndroom of yts, hoe pakt dat dan út? Dan út? komt it allegear klear? Want inderdaad, ja, hoe sjocht syn takomst derút? Sis it. It is echt in bytsje wol wat de tiid ús leare sil, tink ik. Hè, ik hoopje natuerlik dat hy sa gewoan mooglik grut wurdt en mar ja, dat moat ek noch blike, omdat we dus net sa goed witte hoe't hy him fierder ûntwikkelje sil.
Nee, nee. En hy hat allinnich it syndroom fan Down? Of hat er ek noch oare beperkingen derby?
Nee, nee, fierder net dat wy witte teminsten.
Nee, hy hat gjin, ek net medyske beperkingen sis mar? Hearst wol faak dat se dan ek wol problemen mei it hert hawwe, of
Ja, dat uh, ja, dat wol, mar dat is inderdaad wol, ja, veelvoorkomend.
Ja, ja. Dus hy hat wol wat ekstra medyske oandacht nedich.

Nee, nee. Dus dat is allegear wol ûnder kontrôle op it stuit, ja. Dus en jim wolle dus graach noch in twadde berntsje, mar ja, dat leveret ek wer in hiel soad fragen op.
Ja, want ja, wat, je ha tsjintwurdich natuerlik wol allegear ûndersiken, mar uh, ja, no ja, wat dogge je dan natuerlik as je der wol achterkomme dat in berntsje wol wer wat hat?

En, dus ja, wat dogge je dan? Gokke je it derop en dan op hoop dat it goedkomt en dat hy aansten in hiel stabyl leven toch wol uh, temjitte giet? Hè, want as hy ek sa mei spul smyt en, no, stel, je ha in popke te lizzen yn dyselde keamer, no ja, dat, ja.
Ja, dat is inderdaad wol yts wêr't je dan wol even oer neitinke, ja.
Ja. Of, ja, dus in twadde berntsje mei uh, no, yts fan in, no ja, beperking of handicap ofsa op 'e wereld sette, ja, dat is ek net wat je wolle.
Hè? Mei de earste dan gebeurt it je en de twadde dan tinke je fan, ja, en dan witte je al in bytsje wat, ja, wat it allegear ynhâldt en dat is, ja, dat leveret wol ekstra fragen op, ja.
No ja, ja, want it is wol wat in dilemma, hè, wêr dogge je dan goed oan? En uh, ja, kinne je dat, ja, is der, sit der yts erfliks ofsa?
Ja, want is dat alris ûndersocht? Oft der ek erflike komponinten binne by jim? Of?
Nee, dat ha we fierder noch net, no ja, echt nei sjoen, omdat we dus earst tochten fan no, we moatte earst mar even, no ja, we sjogge de oankommende pear jier even sa, en dan sjogge we letter wol oft we noch wol of net in twadde berntsje wolle.

Nee, dat wie ek echt, want dat wisten we ek net fan te foarren.
Nee, ik soe sizze, wisten jim it fan te foarren? Mar dat is dus net.

Nee. Dus dan kinne je dêr ek net per se op foarbereide en, no ja, miskien dan wol wat nayf west, mar uh, ja, no mei in twadden, wurde je dêr ekstra allert op sis mar. Dus dan uh, ja, wolle we it wol goed dwaan. Mar ja, wat is dan goed? En wat is dan ek ferstannich om te dwaan?
Ja, no ja, ik wit wol, dat se kinne wol bepaalde testen dwaan uh, dus dêr soene jim miskien yn it sikehûs nei ynformearje kinne. Ik tink, uh, no, ik tink hast dat jim eigen arts miskien it bêste noch foar trochferwize kin ek. Dus uh. En, wat ek kin, hast bijvoorbeeld ek in hiele moaie website foar âlders mei bern fan syndroom fan Down en dêr stiet ek in hiel soad ynformaasje op. Dus dêr soest ek ris even op sjen kinne, want ja, dat, dat erflike stikje, dat giet myn pet ek te boppe. Dat wit ik ek net presys hoe't dat allegear wurket, natuerlik. Mar do hast wol uh, no ja, dêr kinne se echt bêst in soad ûndersiken kinne se dwaan. En, uh, no ja, kinst sowieso foar dysels ek ris even op dy website sjen, want uh, dêr stean bijvoorbeeld ek wol oare âlders, no der binne mear âlders dy't natuerlik mei itselde dilemma worstelje. Dus dan kinne je ek ris in kear, no ja, miskien in kear wat ferhalen lêze fan oare âlders en der binne ek wol kontaktgroepen, ek hjir yn it noarden wol, dat je mei oare âlders ek, no ja, kontakt ha kinne oer bepaalde ûnderwerpen. Dus dat soe miskien bêst helpe kinne yn dit gefal, om ek ris in bytsje inzage te krijen fan ja, hoe giet dat dan. En miskien binne der ek wol oare âlders dy't wol twa berntsjes mei in beperking hawwe, no, dat je sjen kinne fan no ja, en hoe dogge dy dat dan. Dus dat je ek op dy manier uh, no ja, dat je gewoan ris sjogge wat der allegear is en, ja, it dilemma sels wurdt der net oars fan, tink ik, mar it kin wol helpe yn de keuzes dy't je dêryn meitsje, tink ik, ja.
No ja, inderdaad even hearre fan wêrom oft sommige minsken de keuze makke ha om wol inderdaad in twadde berntsje of net, dêr binne je dan ek wol benijd nei, ja, ja. Fan uh, wat dan foar hun, wat it foar hun de ôfwaging makke, sis mar, hè. Want ja, wy komme der no sa noch net út sis mar, we ha ek net genôch om ôf te wagen, mar ek, ja, wy ha noch wol wat paadsjes natuerlik dan te berinnen inderdaad, by de dokter, en hjir, ik wit ek net hoe lang oft soks dan duorret.
Nee, dat wit ik ek net, hoe't sa'n erflikheidsûndersyk der útsjocht, hoe lang oft dat duorret, dat is, nee, ja, inderdaad, en oars inderdaad, yn 'e zwangerschap dogge se natuerlik ek testen, mar ja, dat is wol foar jesels, ik tink wol dat je dat fan te foarren foar jesels hiel goed witte moatte fan, uh.
No, dat is ek it lêstige, hè, wat ik sei, uh, ja, dat fyn ik ek it lêstige om te sizzen fan no, dan litte je it fuorthelje, want ik tink net dat dat, ja, dat giet dan sa tsjin je gefoel yn, ek omdat je no al, hè, ûndanks dat hy ek in syndroom hat en ik soe it in twadde berntsje net gunne, mar it is wol je bern.

Hè, dus dat, uh, en ek al is it dan noch net, net op 'e wereld, dan is it noch steeds wol je bern. Hè, dus dat uh.
Nee, dat is, dat draait dan wol tsjin je gefoel yn. Uh, ja.
Ja, presys. Dus dat is ek, ja, kinne we dan better, ja, in oare wei dêrop ynslaan inderdaad, mar ik tink dat ik dan by de arts even.
Ja, dêr soe ik echt even in kear, dêr moatst echt medyske help by ha gewoan, want ja, dat giet ús pet ek te boppe. Mar uh, dat is wol, no ja, wol goed om, no ja, mei alle dingen dy't al spylje is dit natuerlik ek wer in fraachstik en ja, je wolle op in gegeven momint ek uh, no ja, hoefolle fragen kinne je op in dei hawwe, no. Dus dat is, ja, nee, dêr kin ik wol foarstelle dat it fijn is dat je dêr ek ris in bytsje wat mear uh, no ja, help by krije om te sjen fan ja, wat is dêryn mooglik.

En uh, ja, wat kin no en wat moat letter.

Ja, nee, dat is inderdaad, no ja, dêr ha je dilemma's, dus uh, begryplik. En uh, even sjen, wat ha we noch mear nedich oan ynformaasje. Want uh, no ja, we ha it foaral ek oer skoalle hân, want dat is wol ien fan de grutte dilemma's as ik it sa, no ja, as ik it sa eventsjes gearfetsje mei, dan is dat wol ien fan dyn grutte fragen, fan ja, hoe moatte we mei skoalle. Kin hy eventueel wol nei de folgjende groep. Net nei de folgjende groep. en. Hoe sjocht syn takomst der op skoalle út, sowiieso.

Ja, ja. En noch in fraach dy't ik hear is fan ja, hoe gean wy thús it bêste mei him om? Hoe kinne we thús, as er in kear lilk is, hoe kinne we dat it bêste oanpakke? Wat is dêr handich yn? Wat kinne we better wol, wat kinne we better net? Better net? uh, en dêrneist is it ek bêst wol, no, watst oanjoust, fan no, we ha thús natuerlik ek wol de dilemma's fan, no ja, man is der jûns pas en dan is hy wierskynlik al, no ja, yn hiel folle gefallen al op bêd. Dus hy snapt soms net helemaal wat der dan oerdei gebeurd is. Dus uh, no ja, dus dêr is ek noch in stikje fan, no ja, hoe kinne je hjir tegearre ek mei omgean? Hoe kinne je tegearre dêr ek yn oplûke? Want dat is, tink ik, wol hiel belangryk en as ik dy goed hear, wolle jim dat ek wol hiel graach, om dêr tegearre, no ja, mei syn twaën in soad plan foar te meitsjen en mei syn twaën dêr ek foar te gean. Dus uh, no ja, en, uh, no, en wat ik ek hear, is dat jim winsk foar eventueel noch in twadde berntsje, wat uh, dy't der wol seker is. Ja, en, uh, no, en wat ik. Ja, no ja, wêr't jim wol ek de nedige fragen by hawwe, want ja, dat hat ek bêst in ympakt op jim gesin, wêr't natuerlik ek al in broer dan is mei uh, dy't ek ekstra oandacht nedich hat, en ja, yn hoefier kinne je dêr sels, no ja, yn hoefier is dat erflik, ja.
Ja. En inderdaad, is it ferstannich om dat, ja, uh, om dat te dwaan, of helje we dan tefolle, ja, ûnrêst út sis mar ek thús, hè?
Ja. Ja, ik snap de ôfwaging, mar it is inderdaad ek wol wer lêstich, want ferstannich, ja, dat is hiel yngewikkeld natuerlik en dat sil niemand oan jim fertelle kinne, oft it ferstannich is of net, tink ik. Dat is in keuze dy't jim sels uh, toch úteinlik aansten in kear meitsje moatte, mar wat wol kin, is soargje dat je in hiel soad ynformaasje hawwe, dat je wol foar jesels dêr in keuze yn meitsje kinne foar it gefoel yn ieder gefal.
Ja, presys, dat we, ja.
Want ja, it is inderdaad, om te sizzen ja of nee, dat giet in oar net foar jim dwaan, dus dat uh.
Nee, mar, hè, dat kinne we dan inderdaad wol ôfwage mei de uh, mei de kennis dy't we dan eventueel allegear ha.

Mei de tiid, dus uh.
Ja, nee, mar dat uh, dan uh, dan ha ik foar myn gefoel wol aardich de fragen boppe tafel tink, of hasto noch dingen wêrfanst seist fan no, dit ha we no noch helemaal net besprutsen en uh?
Nee, ik tink uh, dat it foarearst sa wol uh, wol dúdlik is, dat we sa wol in hiel ein komme.
Ja. Want dan uh, no, dan gean ik dus soargjen dat we kontakt opnimmen gean om op skoalle dus mei te sjen, wêrby se gean sjen fan ja, hoe giet it op skoalle yn it gedrach, mar ek yn uh, no ja, hoe kin hy meikomme mei de lesstof en ek it stikje taalûntwikkeling, wêr de fragen oer binne. Dus dan, no, dan gean we dat dwaan. En uh, no, ik sil dij noch eventsjes wat uh, linkjes stjoere fan uh, no, bijvoorbeeld fan de website foar de ynformaasjes foar âlders mei bern mei it syndroom fan Down en uh, no ja, dat soart dingen kin ik even mei dy diele.

En der is fêst wol mear te finen, mar ik sil even yn ieder gefal even diele wat ik ha en dan kinst dat, no ja, kinst dêr miskien noch wat ekstra ynformaasje krije, of miskien wol kontakt mei minsken krije dy't uh, mei deselde pine worstelje. En uh, no, en dan moatte we gewoan noch even sjen hoe dat, wat der fierder út dat, no ja, wat fierder earst út dat ûndersyk fan skoalle útkomt, en dan, ik tink wol dat it dan dêrnei ek handich is, dat der gewoan ek eventsjes ien uh, mei komt sjen fan hoe giet dat dan thús en uh, no ja, en hoe kinne jim dêr de help yn krije dy't dêrfoar nedich is, om dêr gewoan sels ek mei om te gean. Want it is uh, oars komt der wol in hiel soad op dyn bordje telâne en dat, no ja, it is no inderdaad fysyk noch te dwaan, mar dat wolle je net tot hiel lang dwaan, nee.
Nee. Nee, dêrom.
Nee, dat begryp ik. No, dan ha we folgens my sa wol in aardich plan lizzen. Dan gean we dat útwurkjen en dan gean we dêrmei oan 'e gong en dan uh, hooplik dat we gewoan uh, derfoar soargje kinne dat hy hartstikke fijn dêr in pear stappen foarút dwaan kin en dat it jim ek helpt.
Ja, dat soe moai wêze. Ja, dêr bin ik benijd nei. Ja. No, bêst. Hartstikke bedankt.
Dogge we it earst sa, oké.